Dan draai ik de laptop even om, dan kinsto dy brûke.
Ek noch even ynkomme, foardat

En oars ha we even pauze.
Sa is it. Gean jim gong, soe ik sizze.
Oké. No, wolkom. Do bist troch de húsarts ferwezen nei my. En uh, omdatst wat lêst hast fan bepaalde klachten. En hjoed gean we tegearre sjen fan goh, wat spilet der by dy. Wat is der eigentlik oan 'e hân? Uh, gean ik dwaan troch dy in soad fragen te stellen oer no, wêr'tst wat wêr'tst lêst fan hast. Uh, en dan gean we fan dêr út tegearre sjen wat we dêrmei kinne. Der is ek alle romte foar dyn fragen, dus stel dy ek foaral ast se hast. En uh, dat is in bytsje hoe't it der hjoed útsjocht.
Ja. Ja. Nee, ik hie al even belle mei, ik tink dat it in assistint fan dy wie. Nee, ik ha, ik ha foarrich jier in hiel swier ûngelok hân. Ik wie mei de auto oan it riden gewoan by ús yn 'e buert, op sa'n tachtich wei. En toen ha ik in freeslik ûngelok hân. Gelokkich, de oare minsken dy't der yn sieten binne der allegear goed fan ôfkaam. Ik ha sels, ha ik der swier ûnder te lijen hân. De auto kaam fan links, ik ried sels no ja, nei in krúspunt ta en hy hat my folledich rekke. Ik ha toen ek in hiel skoft yn it sikehûs lein, sels yn koma west.

Uteinlik bin ik dêr goed fan ôfkaam. Uh, ik bin dêr útkaam en no, dêr binne we ek allegear hiel bliid om, mar uh, it is noch wol, no ja, ik merk yn gewoan, yn alles, as ik moarns al wekker wurd nei in slechte nacht sliepen, want no ja, it komt, it komt toch noch wol faak omheech.
En wat merkst dan oan dysels op sa'n momint?
Dat it gewoan, it is hiel lêstich loslitten. Ik kin, ik kin, as ik der even by weigean, dan komt it altyd wer werom. As ik dan jûns op bêd lis, dan, no ja, dan begjint it yn ien kear wer fan ja, it hie ek hiel oars gean kinnen. En dan komt eigentlik dat hiele momint wer nei foarren.

Ja, en dan sit ik soms te triljen yn bêd en no ja, dan sit ik rjochtop yn bêd, moat myn frou der ek hast by komme, sa, dan komt it soms allegear wer omheech.

Dat, dat momint dat je dy auto op je ôf sjogge en dan ek noch dat der minsken neist je yn 'e auto sieten of, dat wie wol in hiel swier momint foar my. En no ja, dat merk ik eigentlik yn alles wat ik doch.
Sorry, wêr fielst it dan?
No ja, ja, it is gewoan, it is altyd oanwêzich. En dan, af en toe ha ik dan ek hertkloppingen yn 'e kiel. En dan, ja, dan wurde je der ek hiel bewust fan.
Ja. Dus ik hear dy sizzen, ik ha hertkloppingen, folle spanning yn dyn liif op sa'n momint. Mar do sjochst it ek foar dy yn gedachten?
Ja, en dan, ja, dan moat ik echt gewoan even, dan gean ik op it balkon sitten nachts hear. Dan moat ik even frisse lucht ha.
Dan giest der echt even út.
Ja, ja. Wy wenje gelokkich tsjin it parkje, dus dêr, no ja, dêr hearre je of sjogge je ek gjin auto's. Dus dat skeelt hiel folle. En ik set ek faak gewoan, no ja, dan gean ik even in natuerfilm ofsa sjen.

Dan moat it gewoan even, even ôfstân.

En dat wurket wol hiel goed.

Ja, dan, dat, de iene dei is it frij goed, oare dagen uh, is it hiel swier. Dan, no, by it hearren of by it foaral toetsjen ofsa, dan, dan no ja, dan komme eigentlik dyselde symptomen wer.

En kinst my ek ris meinimme nei wat der dan, watst dan foar dy sjochst yn dyn holle? Kinst dat útlizze?
Ja, it, ja, ik wit der sels ek net mear safolle fan it momint fan. Want it is, it is eigentlik sa gau gebeurd, dat ik it uh, dat ik it my eigentlik my net foar de geast helje kin. Allinnich dat momint dat dy auto op my ôfkaam. Wat dêrnei gebeurd is, dat is by my hielendal swart.
Dus do sjochst him dan eigentlik op dy ôfkommen en dêr hâldt it op.
En eigentlik it gefoel dat it oeral gebeure kin.

Dat, no ja, dat, dat bliuwt by my.
Ja, it is dy kompleet oerfallen, sa'n momint. Ja, ja.
Ja. En it kin út elk, it kin achter elke hoeke weikomme no. En dat, no, dat fyn ik lêstich.

No, ik trilje der hast oer, ik fyn it ek lêstich. Thús prate we de wol oer, mar ja, de bern binne der ek by. Uh, no, dat hat ek prioriteit en dan falt it der soms ek wat neist en dan is it pas jûns dat it wer weromkomt.

En dat, dat bliuwt noch lêstich.
Ja, want fielst it oankommen, of is it derynienen? Dy klachten dy'tst dan hast?
No, sjoch, dy klachten, dy binne eigentlik fanôf it begjin der west.

Mar as ik sa'n momint ha, dat dy symptomen echt, no ja, no ja, ik ha ek wol minsken sein, dy sizze ja, do hast in oanfal. Wat ik dan krij, dan, no ja, dan, dan hoecht der mar ien, ien knipper te wêzen, of it is in auto, it is ljochten, dan, dan komt it wer werom.

Ja, it is, no ja, sjoch, nachts, dat minne sliepen. Ja, en dat lûkt him eigentlik troch oerdeis. Ja, dan moarns al lêstich opstean, fierder bin ik ek hiel beperkt yn wat ik no dwaan kin omdat ik, omdat ik it gewoan hiel lêstich fyn om nei bûten te gean. Dus dan, dan komt myn frou, myn bern dy helpe my faak, mar ja, dy ha ek net altiten tiid. Dus ja, dan komt ek wol wer, dan hinget it ek fanôf, ja, dan kin ik net mear. Ik wie froeger in fanatyk fytser, dat kin ik ek al net mear dwaan. Ja, en dan gean je ek oer jesels neitinken. Dus dat fyn ik ek wol dreech, ja.
Ja, ja. Want do seist, ik fyn it eigentlik wol lêstich om nei bûten te gean, dêr sit al in drompel foar dy.
Ja, ja. Ik moat eins altyd minsken om my hinne ha.

Ja. En fytsen dochst ek net mear, watst altyd graach diest, omdatst dan yn it ferkear bist.
Ja. Dan moat ik, dan moat ik ek echt ien by my ha, ja. Want ik, no ja, allinnich op de fyts stap, foaral doarp of stêd yngean, dat, nee, dat sjoch ik lang net sitten. Nee.
Hast al wer ris yn in auto sitten?
Ik ha, ik bin af en toe ris brocht, mar dat befalt my, dat fyn ik ek noch lêstich. Ja. Dan moat ik soms wolris hast de eagen tichtdwaan, sa, sa tichtby komt it dan yn ien kear wer. Ja, en sjoch de trein, dat is allegear rjochtút, dat giet noch wol. Uh, bus kin ik ek noch wol, as ik net te fier foaryn sit, mar it autoriden sels, dat, ik wit net oft ik dat oait wer kin. Nee. Dat, dat is noch sa fier fuort. Ja, dan kin it ek, sjoch, it lêstige is, dan kin ik sels ek yn dy auto's, dan kin it yn ien kear allegear wer omheech komme. Dan ferlies ik gewoan gau, no ja, hast de kontrôle dus.
Bist dan ek uh, do seist, as ik yn 'e auto sit, kin it wer weromkomme. Bist dan ek bang datst op sa'n momint dy klachten krijst? Dat se der noch net binne, mar datst se krije kinst?
It is, it is de eangst foar eangst eigentlik.

Want dy eangst dy, ja, dy fiele je op, dy eangst fiele je as je sa'n, no ja, as it der yn ien kear oankomt, as je dy oanfal ha.

Mar ek de eangst dat dy oanfal komt.

Dat krëarret eigentlik in, no ja.

Ja, do sitst in bytsje yn sa'n sirkel inderdaad, ja.

Nee. Dus do bist bêst in protte oan dyn hûs kluisterd.
Ja, dat fyn ik wol, dat, dat jout je in hiel oar leven.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

Dat kin ik noch in protte fanút hûs dwaan. Ja. Mar ja, dan, de kollega's sjogge je al minder, dan binne je net by de fergaderingen derby, dan uh, omdat je al minder bûten komme, ja, mis ik ek dy ferbining. Ja, en dat fyn ik ek wol hiel spannend, want ik wie der altyd wol foar myn wurk. En dêr gie ik altyd mei plezier op 'e fyts ek hinne.

In protte ek mei kollega's oerdeis dingen dwaan, in rûntsje rinne, dêr helle ik ek wol in protte fan myn, no, plezier en it is toch in grut diel fan je leven, dus ja.
Ja. En hast it idee dat dyn sosjale kring eigentlik lytser wurdt op dizze manier?
Ja, ja. Ja, ik bin wol hiel bliid dat myn famylje der foar my is en myn freonen komme ek wol faak, mar ja, dat is mar, it is mar in beperkte kompensaasje dy't je dêrút helje. En wat ik dan ek wol hiel lêstich fyn, is, ja, ik lit se altyd foar my komme, hè. Ik kin eigentlik niks wer weromdwaan, af en toe in kaartsje skriuwe ofsa, dat lukt my noch wol, of in lyts oar gebaar. Mar yts foar hun dwaan of gewoan thús of by heit en mem yn 'e tún noch even wat dwaan, no, sokke dingen wie froeger, dêr steane je net by stil, dat diene je gewoan. Dat, dat is no hiel lêstich. Dus it feit dat ik iderien foar my opdraaie lit om yts wat, no ja, toch ek wol wer in skoft lang lyn gebeurd is, dat fyn ik ek wol lêstich ja.
Ja, fielst in soart skuldgefoel nei dyn omjouwing ta?
Ja. Ja, sjoch, it is wol yts wat ik, uh, mar ja, úteinlik, dit ha ik, it is eigentlik troch my feroarsake ha ik in bytsje it idee. En no ja, en dat ik sa weinich wer weromdwaan kin, ja, dan fiel ik my wol wat ferskuldige. Dus dêr hoopje ik letter noch wol in protte foar wer weromdwaan te kinnen, as sy oait yn in situaasje komme wêr't se ek, no ja, help nedich ha.
Do seist, it is troch my feroarsake. Hoe sjochst dat?
Ja. No sjoch, dat is dat idee fan dy auto, hè. As ik dat no, as ik dêr twa meter de oare kant op riden hie, dan uh, dan hie it al hiel oars wêze kinnen.

En dan, no ja, dan hie ik der better fan west en dan hiene dy minsken om my hinne dat gewicht ek net op hun skouders om it sa mar te sizzen.

Ja. Mar ja, je begjinne, je begjinne oerdeis te tinken en je hâlde net wer op.

Ja. En dat is dat stikje sliep ek wer, dat hat, dat is gewoan echt, no ja, ik slepte altyd hiel goed en sindsdien, it is, it is noait wer sa west as it wie.
Hast echt nachtmerjes?
Ja, nachts komt it ek omheech, en dat fyn ik noch wol it alderswierste.

Want oerdei, ik lêsde der lêsten ek in stik oer dat je, oerdeis ha je ek wol fantasy, mar nachts is dat noch tsien kear sterker.

Dat is hast asof je dat momint sels wer meimeitsje.

Ja. Dus it binne inderdaad echt in soad flashbacks sis mar nei wat der toen bard is. Ja.
Ja. Ja. En ik fyn it no ek, ja, sa't ik hjir no oer sit te praten, dat hie ik, dat hie ik in pear maand lyn ek al net kinnen. Ik moat my no ek al betwinge dat it net omheech komt en ja, ek mei myn frou in protte, uh, no ja, dêr ha we it wol oer hân, dat it op sa'n momint net gebeure soe. Ja, se koe der hjoed helaas net by wêze, mar oars hie ik dat ek. Ik bin gelokkich yn goede hannen hjir, mar nee, dat, dat bliuwt lêstich.
En jo sizze, ik moat my echt, ik moat it echt tsjinhâlde. Hoe dochst dat?
Ja, dat is, dat is dy ôflieding sykje. Wat ik nachts ek doch, dat ik op it balkon sitten gean, dat ik even wat natuer sjen moat, dat, no ja, dat wol de holle derôf helpe, ja.

Ik ha se, ik ha in hiel skoft yn koma lein, dus ik wit net, folgens my toen ik wekker wurde, dat wie allegear, dat is no wat in fage, dêr bliuwt it allegear wat griis by my.

Uh, earst, earst like it wol goed te gean, mar ja, dan freegje se yn ien kear dat it wer, dat je wer fierder geane, en dan, no ja, dat is eigentlik in bytsje in yllúzje dat je fierder kinne, want je kinne net fierder.

Ja. Hast it gefoel of stiest stil, of fanôf dat momint?
No ja, fanôf dat momint, ik bin wol hiel bliid dat ik wer nei hûs ta gean koe en dat ik in protte dingen ek wol wer oppakt ha, want it is net, it is net allinnich slecht, hear, dat lang net. Mar uh, as ik sjoch hoe't it de lêste moannen gien is, dan uh, hie ik graach in stapke fierder west, ja.
Want is dat feroare yn 'e lêste moannen? Is it uh, slimmer wurden, is it better wurden? Wat, hoe is dat gien?
Dat hinget ek wat fan it momint ôf. As der oare dingen yn 'e, yn 'e, thús of yn 'e famylje is, spylje je dan wol, dan kin it yn ien kear hiel bot wêze, mar it kin ek wêze dat it in wike wer wat better giet en no ja, in wike lang. Ik hie lêsten ek, in wike lang, hie ik ek, no, gjin lêst fan kin ik net sizze, mar ik hie net sa'n momint fan oanfal, dat hat my net oerfallen dy wike. Mar dat kin oare wiken wer, no, dat ik elke nacht op it balkon sit om it sa mar te sizzen.

Nee. Dus it is net ast in drokke dei hân hast.
Myn frou hat wolris sein, hâld even in skrift by, fan skriuw der yn op fan, no ja, dizze tsien dingen binne der en hâld even by fan no ja, as ien fan dy faktoaren ek yts meispilet, mar sa bot bin ik der ek, sa bot probearje ik der ek net mei beuzich te wêzen.

No ja, dat is wol, dat yn ien kear wer je oerfalt en je witte net wêr't it weikomt, dat makket lêstich en dat, ja, mei dy eangst derby, is dat hiel beperkend.

Dat fyn ik hiel muoilik.

Ja. Ja, hé, en do seist, ik bin wol wer oan it wurk, ik kin fanút thús wol wat wurkje. Hoe giet it mei dyn konsintraasje?
Uh, ik wurkje no dieltiid. Uh, ik, ik, net sa yntinsyf as ik earder die. No, op it wurk sels, ik wurkje by de provinsje. Provinsje, se binne der wol hiel goed, se stean der hiel iepen foar om my temjitte te kommen. Uh, ik bin mei lytse dinkjes begûn. Ik wurkje no ek, no ja, in pear oeren per dei en ik mei it dellizze wannear't ik wol. Dus ik ha dêr de frijheid yn krigen dy't ik ek wol nedich ha. Ha, oan de oare kant merk ik ek wol dat ik, no ja, af en toe wol langer trochgean dan ik eigentlik trochgean moat of wol. Want ik fyn it lêstich om lang in taak te hâlden, mar dan wol ik it wol ôfmeitsje.
Oh ja, dus dan setst wol troch.
Ja, en dan, dat is ek, myn frou hat ek wol sein, dat is af en toe ek kompinsaasjegedrach, dat ik wol sjen litte dat ik it wol kin. Uh, ek omdat oare minsken om my hinne, no ja, safolle foar my dogge, mar uh, no ja, om tsjin dy, eigentlik tsjin dy konsintraasjeproblemen yn te gean, probearje ik soms noch hurder te gean. En dat, no ja, sa spilet it eigentlik yn je hiele dei troch.

En dat fyn ik wol, no ja, dat makket it gewoan hiel oars.
Ja. Hé, en ast dat dan dochst, hè, do seist, ik set wol troch want ik wol it graach ôfmeitsje. Hast dêrnei ek mear klachten sis mar ast dan stoppest mei wurkjen? Fielst, fernimst dêr wat oars oan?
Ein fan 'e dei kin ik dan wol, kin ik dan wol frij duzelich wêze. No ja, lichthoofdigheid, dat hie ik eartiids ek wol.

Uh, mar dat wie al in hiel skoft better, ek troch dat sporten, dat fytsen ensa, dat holp my ek wol in protte. Uh, mar ik ha soms wol it idee dat ik, no ja, dan bliuwt it echt draaien om sa mar te sizzen, yn 'e holle. As ik dan jûns lizzen gean, dan moat ik echt, moat ik echt de tiid nimme.

Ja. En do seist, ik gean der nachts wolris even út, sit ik even op it balkon, of ik sjoch even nei de natuer, in natuerfilm. Hast oare dingen probearre om te sjen fan hé, oft dat de klachten ferlichtet?
Ja. Ja, wat ha je net probearre? Oerdeis probearje je fan alles, alle lytse dinkjes om it better te meitsjen. Mar echt, no ja, echte struktueren of oare dingen, nee, dêr ha ik my, dêr, no ja, dêr ha ik ek noch net genôch romte foar hân om dêr, no ja, mei, no ja dêrfoar bin ik hjir úteinlik ek, om mei jim dêr in plan op te stellen. Want ja, dit moat úteinlik, moatte je toch wer in bytsje yn goeie banen libje.

Ja, dus ik ha, ja, ik siet ek altyd wol, no ja, dat seit myn frou dan ek, dat ik oan 'e fitaminen moat, want no ja, mar dat hat ek net in protte holpen, nee. Nee, ik kin eigentlik net sizze dat dat yts útmakke hat.

En no bist hjir, en hopest om samen te sjen fan hé, wat kinne we dwaan om dy klachten dy'tst erfaarst wat te ferlichtsjen?
Ja. Ja.

En as ik it dan even, even allegear by elkoar pak, hè, dan, dan is it, goh, ik ha in swier ûngemak hân, ik ha yn koma lein. Uh, eigentlik fanôf it momint datst wer nei hûs ta giest, kamen dy klachten wat opsetten, hè, fan.

Dat ik eigentlik, eigentlik ha ik dy fraach ek al fêstgrepen, no ja, foardat ik it eigentlik al hie.

Ja, en dan hear ik dy sizzen, goh, ik, it sit my eigentlik altyd yn 'e holle en yn myn liif, ik fiel hertkloppingen, ik fiel my soms duzelich, hear ik dy sizzen. Sliep slecht, nachtmerjes, it komt af en toe wer werom, dan sjochst it echt even foar dy, dat dy auto op dy ôfkomt.

Do komst eigentlik folle minder dyn hûs út, want dan moatst it ferkear yn en dan, yn sommige gefallen slagget dat al, hè, ast mei de trein kinst, mar foaral as der mar ien by dy is.
Ja. No, ast it sa seist, ja, ik fyn it wol
Ja, docht it wat mei je?
En dan tink ik wol fan ja, hast in jier lyn is it gebeurd en dan hoopje ik dat alles gebeurd is, mar ja, it bliuwt mar achter dy oan kommen.
Ja, ja. Ja, en ek, dat is net in rare, eigentlik hasto in, is it gewoan in hiele natuerlike reaksje fan dyn liif op in hiel stressfol momint, hè, op it momint dat dat ûngemak gebeurde, dat dy auto op dy ôfkomt. Op sa'n momint fiele je yn je liif fan hjir stiet wat te gebeuren.
Dat flechtgefoel, dat, dat.
Dat, ja. En dyn.
weigean, mar dat giet mar net fuort.
Nee, want dyn liif bliuwt eigentlik in bytsje yn dy stand hingjen, dus dy hiele natuerlike reaksje dy't dyn liif hat op sa'n momint, uh, dy, dyn harsens, dy hâlde dat eigentlik fêst.
Ja. Mar is dat, is dat nei sa'n skoft, ha je dat noch steeds?
Dat kin, ja.
Want it is foar my al hast, ik bin al in healjier bin ik alwer út dy koma wei.
Ja. Ja, dat kin. Guon minsken dy hawwe dat, dy hawwe dat fuortendaliks, nei sa'n heftige gebeurtenis. Soms ûntstiet it ek pas nei in jier, dat se dan yn ien kear dy klachten erfaren gean en dat noch krije, dat kin hiel bêst, ja, dat is net ûngewoan. Mar it beperkt dy wol hiel bot, hè, dat omskriuwst ek.

Mar binne der ek útsichten fan komt sayts wol wer goed? Want ja, as ik sa dy lêsten moannen sjoch, no ja, dêr ha ik sels net in protte feroaring yn sjoen.

Nee, dat snap ik ek. Ast der sa'n skoft yn sitst, dan sitst eigentlik yn sa'n sirkel. Dan is it ek wol lêstich om te sjen fan hoe stappe je dêr wer út? Mar dêr binne wol manieren om dêr wer út te stappen, dus dat, dat is it goede nijs. Mar dat is wol in wei ek om te gean, hè, en dat freget ek wat fan dij. Uh, ek datst in hiel goede stap setst troch hjir te sitten.
Ja, mar eigentlik, dit falt my ek swier hear.

En ek hiel lêstich om te dwaan.
Ja, ja. Mar sitst hjir wol. Dus dat is al in moaie stap en uh, der binne ferskillende manieren wêryn't wy dy helpe kinne hjirmei. En sa'tsto dyn klachten omskriuwst, uh, past dat hiel bot by wat wy neame in posttraumatische stressstoornis, of posttraumatyske stresssteuring. Uh, en dêr falle eigentlik presys alle klachten dy'tsto omskriuwst, falle dêrûnder.
Ja, en wat wurd, wat wie it dat no? Wat betsjut dat?
Posttraumatische stressstoornis.

En nei dy gebeurtenis ûntstiet, bliuwt dyn liif eigentlik yn dy stressstand stean. Dy klachten dy'tsto omskriuwst, dy passe hiel bot by sa'n, no sa'n fjochtreaksje fan dyn liif op sa'n momint.
Mar no ja, ik fiel wol, it is net allinnich stress wat ik fiel. Dat it sa ek wer weromkomt. Ha jo dat wolris meimakke?

Want dyn liif, dyn harsens bliuwe it eigentlik hieltyd wer weromheljen en ek as der helemaal niks, ek as wy, sa't wy hjir sitte, kin it sa wêze dat dyn holle dat gewoan hieltyd wer weromhellet. Dus dy hersenen, dy bliuwe eigentlik in bytsje yn de ferkearde stand, yn dy stressstand fan dat momint hingjen.

En dêr kinne we mei oan 'e gong.

En dêr binne ferskillende manieren wêrop't we dat dwaan kinne.
En wêr soe dat dan út bestean bijvoorbeeld?
Der binne wol ferskillende opsjes, mar ik tink dat it belangryk is, uh, do kinst al hiel goed omskriuwe watsto fielst yn dyn liif, hè, op sa'n momint en ik hear dy ek sizzen, probearje it te ûnderdrukken. Mar eigentlik is it momint datst al fielst fan hé, der komt wat op, soene we mei mekoar sjen kinne oftst bepaalde bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen dwaan kinst, of ontspanningsoefeningen dy't dy op dat momint helpe om dat gefoel wer wat kwyt te reitsjen. En der binne ek ferskillende manieren, dêr kinne we samen nei sjen, wat der it bêste past by dy. Uh, om dy gedachtes dy't dyn holle, dyn hersenen eigentlik kreëarje oer dat momint, om dy in bytsje, uh.
In plak te jaan ofsa.
Ja. Ja, en miskien, ja, it klinkt wat nuver as ik it sa sis, mar miskien in bytsje te herprogrammeren, hè, want dy hersenen bliuwe dat, dat gefoel oproppen.

Ja, kloppet, ja. Hè, dan kinne we bijvoorbeeld sjen nei EMDR, dat is in bepaalde terapy mei in hiel muoilike Ingelske namme. Uh, dy giet oer uh, dêryn freegje wy dy eigentlik om dat momint wer yn dyn gedachten te nimmen. Dat is bêst pittich, hè, dat fertelst ek, ik fyn it eigentlik wol hiel lêstich, it leafst doch ik dat fuort.

Mar tidens dy terapy probearje we dat krekt wat nei foarren te heljen en wylsto dêr oan tinkst, uh, giet der in ljochtje steeds hinne en wer of dogge we mei fingerknippen en dy moatsto folgje. En dan hat dyn holle it eigentlik hiel drok mei én tinke oan dat ûngemak, mar it wurdt ek ôflaat troch dy bewegingen dy'tsto dwaan moatst. En op dy manier kinne dyn hersenen net ek noch dy stressreaksje jaan en leare dyn hersenen fan hé, ik kin hjiroan tinke sûnder dat ik dy stressreaksje haw.
Dan, no, kinst dat noch in kear sizze? Dan tinkst eigentlik dat ik, dat ik dat troch oernij mei te meitsjen, dat ik dat fuortkrije kin?

En dat, dan kinne dyn hersenen, dyn werkgeheugen wurdt dan eigentlik in bytsje overbelast en uh, dat tinkt dy, oh, mar ik kin no net én dy stressreaksje én hjir, dat past net by elkoar, want ik moat ek dy dingen. En dan leart dyn hersenen fan oké, ik hoech dy stressreaksje eigentlik helemaal net te jaan by dy gedachtes.

It is ek net nei ien sesje datst tinkst fan oh, no bin ik der helemaal fan ôf. Dat kostet soms wat mear sesjes, en foar de ien wat mear as de oar. It is wol pittich, mar we witte dat dat by dit soart situaasjes wol goed helpe kin. En dat dat nei in oantal sesjes echt wol lichter wurdt, datst dan tinkst fan oh ja, ik fernim dêr wol wat yn.
Ja. En binne der ek minsken wêr't ik mei prate kin? Dy't dat ek in kear meimakke ha?
Ja, der binne bijvoorbeeld groepen mei minsken dy't deselde uh, soart klachten hawwe. En soms by oare oanlieding, mar wol itselde type klachten.
Want dat seine se yn it sikehûs ek al, doe't ik krekt út dy koma weikaam, fan as der dingen opkomme, dan moat, dan stean der altyd minsken paraat. En ja, je binne net de earste.

Dat soe kinne.
Ja. En wêr bestiet soks dan út, wat dogge je dêr dan?
No, dêr diele je eigentlik de erfaringen uh, sa't je dy meimeitsje. En do, hè, do fregest my fan goh, komt dit faker foar en binne der mear minsken mei? Mar dêr hearre je it eigentlik fan goh, ik bin net de iennige dy't dit erfaart. En dat helpt ek al hiel bot, hè.

Want ik hearde dy ek sizzen fan goh, je gean ek wat oan jesels twiveljen en je eigen byld feroaret dêr wat mei. En yn sa'n groep hearre je eigentlik fan goh, mar der binne mear minsken dy't hjir, dy't hjirmei te krijen hawwe.
Ja, dy't je begripe fan ja, Ja, ja.
Ja, dus dat, dat kin seker helpend wêze. We kinne ek noch sjen nei in foarm fan uh, kognitive terapy en uh, dêr sjogge we ek hiel bot nei welke gedachtes hasto by it ûngelok, welke gedachtes hasto oer dysels? Hè, want do seist, ik fiel my ek minder en it docht yts mei je eigen byld. No, welke gedachtes hast dan op sa'n momint? Hè, dan gean we dêr mei mekoar nei sjen. Uh, en dan gean we ek sjen fan goh, hé, hoe realistysk binne dy gedachten en kinne we dêr ek yts oars tsjinoer sette?

Dus dan probearje we eigentlik dy muoilike gedachten dy'tst hast wat te feroarjen nei wat mear helpende gedachten.
Ja. Ja. Dus watsto seist, eigentlik moat ik my mear, no, dat wie mei dat oare ek al sa, dan moat ik eigentlik, ik moat it in plak jaan, ik moat it júst net fuorttriuwe, ik moat it, ik moat it op ien of oare manier wer oars foarmje.
Ja, no, sa omskriuwst it tink ik hiel moai. En dat, dat is helemaal net sa maklik, want sa is it gewoan ek. Uh, want der wurdt dy wol steeds frege om ergens hinne te gean wêr'tsto eigentlik leaver wei bliuwst, hè, dy gedachtes hasto leaver net. Uh, mar it kin wol hiel helpend wêze om op dy manier dy gedachtes en dat watsto fielst en meimakkest dêr te feroarjen.

Ja. Ja, en dan soe ik wer in bytsje myn leven wer werom, want sjoch, ik sit ek noch wat mei, dat is wer, dat is oan 'e iene kant, dat momint sels, om dêrmei, dy stress fuort te nimmen, mar it is ek uh, dat sliepen en dy konsintraasje ensa. Binne dêr ek dingen dy't ik fuort dwaan kin? Binne dêr, want sjoch, no ha we it foaral hân oer prate ensa, mar kin ik ek noch dingen nimme of oare gewoantes oan?
As medisinen bedoelst?
Ja, sjoch, yts om dat momint sels lichter te meitsjen, of dat ik dy symptomen even, no ja, dat ûnderdrukke, dat leaver net, mar gewoan dat it even fuort is ofsa.

PTSS. Uh, dat is altyd, uh, yn gearwurking mei in dokter. Hè, uh, en dat is ek altyd yn samenspul mei in terapy. Want allinnich in pil jaan, dat is net, dat is eigentlik noait, net de oplossing. Dat kin inderdaad de skerpe kantsjes der wat ôfhelje, en dan ha we it oer in foarm fan antydepressiva, hè, dy't ek de eangst oanpakt. Uh, mar dus altyd yn kombinaasje mei oare foarmen fan terapy.

Dus we se soene it dêr oer ha kinne mei in dokter, hè, soms ha je ek wol uh, uh, ja, nimme we dan bijvoorbeeld oxazepam, hè, dat is gau wurkjend en dat kinst pakke op it momint datst echt tinkst fan oh, no ha ik dat even nedich. Mar dat giet wol yn oerlis mei de dokter.
Ja. En dy docht dan, no ja, foar de stress? Of soe dat ek foar it sliepen wurkje?
Uh, der binne ek wol.
Want sjoch, ik ha ek wol earder heard dat oare minsken bepaalde slieppillen of oare, want no ja, as dy nacht al goed is, dan ha ik it idee, dan bin ik oerdei ek skerper en dan bin ik, no, dan ha ik it idee dat ik wat sterker bin tsjinoer dy symptomen.
Ja. Ja, no, slieppillen dy bestean natuerlik, hè, dy binne der ek. Dat is ek yn gearwurking mei in dokter. Uh, dy skriuwe we, dy wurde wolris tydlik foarskreaun. Uh, ek faak ter ondersteuning. Der sit ek in oare kant oan de slieppillen, dus dêr probearje ik altyd yn kombinaasje mei oare foarmen fan terapy dat te dwaan. Uh, dus it soe kinne, ja. Soest it foar tydlik soest it even dwaan kinne inderdaad. Mar yn oerlis mei in dokter, dat is altyd belangryk.
En watfoar perioade ha we it dan kwa trajekt oer? Wat ik eventueel wol, want ik ha wolris heard dat je dan ek sa'n hiel trajekt of plan opstelle kinne, of dat dat foarskreaun wurdt. Watfoar perioade kin ik dan, no ja, yts mear dat leven wer weromkrije wat ik hie? Sjogge we dan oer in pear maanden of in pear jier?
Ja, dat is muoilik yn te skatten, hè, want je witte net hoe't minsken reagearje fan te foarren, hè, op de terapyfoarmen. Uh, út ús eardere ûnderfiningen sjogge we wol dat je seker wol in healjier ûnderweis binne foardat je tinke oké, ja, ik fiel inderdaad, it is feroare ten opzichte fan earder.
In ferbettering ofsa.
Ja, ja.

Dy hat ek de apartste dingen dêr ek meimakke en ja, dy koe dêr ek noait, dy koe dêr net mear oer. Nee, dy hat, dy hat syn leven lang ek altyd noch, no ja, af en toe tink ik ek wol nei, miskien hat dy man úteinlik ek wol itselde hân.

Dat ek eltse kear dat der yts op telefyzje op it sjoernaal wer foar komt, dan, ja, dan wurde er drekt fuortklikt. Dan uh, dan woe hy der ek by wei wêze. No sjoch, no, hy praat no noch steeds net in protte oer soksoarte dingen, mar ik ha, ik ha wol it idee hân dat hy dêr ek froeger, no ja, noch steeds wol in protte mei sit.
Ja, ja. En hat hy ek help hân dêrby?
Mar sjoch, hy hat der destiids noait wat mei dien dus dat. Oan de oare kant fyn ik dat ek wol hiel lêstich om te tinken dat it by my wol better giet. Dat, no, dat sit ek al sa lang by him sa. Uh, en dat is by my no ek al hast in jier sa. Dus ja, dat fyn ik wol hiel, dat fyn ik wol hiel lêstich.

Mar as jo sa sizze fan no ja, der is eventueel wol in, no, in oplossing of dat der yts is om der wol, no, ferbettering dan stean ik dêr, no ja, dan stean ik dêr mear as foar iepen.
Jaseker binne der manieren, ferskillende manieren en we kinne, ik kin dy wat ynformaasje meijaan, datst dy even ynlêze kinst. Datst tinkst goh, hé, hoe sjoch ik dêr sels nei, hè? Uh, we hoege net no fuortendaliks in hiel plan op te stellen dêrfoar, mar der binne echt wol mooglikheden. En as ik dy sa hear, uh, dan tink ik dat EMDR of kognitive terapy dêr echt wol in goeie bydrage oan leverje kin.
Ja. En soest dat ek in kear foar my opskriuwe kinne? Sadat ik dat thús ek nochris opsykje kin.

Want no ja, it is wol, ik moat aanst even wer wat ôfstân ha, dat fernim ik wol.

Ik wurd gelokkich ophelle. Mar dan kin ik der sels ek noch in kear nei sjen.
Jaseker. Ik ha wat folderkes foar dy, dy jou ik dy straks even mei, kinst thús noch even rêstich neilêze. En ast fragen hast, kinst my ek altyd even belje of maile, dat is allegear gjin probleem. Dus dat kin sowieso.
Ja. En ik hie ek noch wat oars. Ik ha, no ja, froeger as ik dan ek wol stress hie ofsa, dan skreau ik ek wol faak de dingen, gewoan even alles opskriuwe. Dat kin sayts hjir ek foar, want no ja, oan de iene kant, dat wie earder ek wol sa, dan wurdt it even, no ja, as ik dan earder, gewoan foar dit allegear, stress hie, dan, no ja, dan tinke je der even goed oer nei en dan ha je soart fan ek even dat, leegje je it wer en dan kinne je it der even helemaal úthelje. Mar ik bin der no noch net oan begûn want dat wie noch in stap te fier, mar soe sayts ek helpe kinne?
Dat kinst inderdaad, kinst it sowieso besykje. Mar ik hear dy ek sizzen, ik fûn it noch in stap te fier hè, it is ek even erfare wat dat docht op sa'n momint, hè.

Ja, en dan tinke je fan wêr einiget dit?

No, soest der miskien even mei wachtsje kinne totdat it momint dat we daadwerkelijk mei de terapy starte en dan soene we it dêr langsum yn oppakke kinne. Hè, as dat yn it ferline wol holpen hat, uh.
Ja, mar dat wiene mar lytse dinkjes en ja, dit is dan toch wol.

Ja. Ja, ik fyn it wol moai om te hearren dat der, no, skande foar dy oare minsken, mar dat ik net de iennige bin dy't, en dat is dan ek wol wer, want sjoch, ik kin ek alles gean googlejen, mar no ja, as je mei soksoart dingen begjinne, dan komme der ek de raarste wurden en fenomenen út. Dus ik bin wol hiel, ja, ik sjoch der wol nei út om ek dy oare minsken te hearren, oft dy ferbettering sjoen ha en dat der ferbettering mooglik is. Dus no ja, dat, dat kin ik, ik bin wol bliid dat ik dat al, dat jout my ek in bepaalde sterkte yn dit gefal.
Dat jout wat fertrouwen yn hé, kin ik wer oars?
Fan ik hoech hjir net yn fêst te bliuwen.

Ja, ja. Hé, en hast no it idee dat we alles wat der by dy spilet al even by d'ein hân hawwe? Of binne der noch dingen wêrfan'tst seist goh, hjir ha we it eins noch net oer hân?
Ik sil ris even goed neitinke hear. Ja, it binne, it binne faak, it binne in protte dingen, mar ik tink eigentlik wol dat we it measte wol hân ha. Ja. Ja, foaral, ja, dat ha we ek al wat besprutsen, mar dat ferkear, dat bliuwt noch lêstich. Ja, miskien moat ik, ja, ik wit ek net oft dêr dingen foar binne, dat je, no ja, eventueel dat ferkear, dat ik dêr langsum oan wenne kin.
Ja, ik tink dat dat ek ûnderdiel fan de terapy is, datsto hiel goed seist, langsum wer oan wenne kin. Do wurdst aanst ophelle troch dyn frou, seist?
Ja, ik wurd aanst ophelle, ja.

Do seachst hjoed al, dan helje we in goeie earste stap, troch echt gewoan te praten oer wat is my no eigentlik oerkaam, wat gebeurt der by my? Troch dêr faker oer te praten, silst ek merke dat dat langsumerhân makliker giet, hè, om dat gesprek te gean yn kombinaasje mei de terapy dy't we ynsetten gean. En dan is it ek stap foar stap, uh, en eigentlik hear ik dy dat ek wol in bytsje sizzen, dochst dat ek al wol in bytsje. Toch stap foar stap wer wat werom yn it ferkear. Uh, en troch earst mar ris yn 'e buert fan auto's te wêzen, want do stapst der no wol yn omdat dyn frou neist dy sit. Dat binne eigentlik al hiele moaie stappen.

En dat kinne je langsumerhân wer in bytsje útbouwe. En uh, of troch langsum in blokje te gean rinnen, uh, wêr't wol mear ferkear is, hè, want no ûntwykst dat noch in bytsje. Uh, mar dat binne hiele lytse stapkes. Steeds in bytsje mear op te bouwen en datst steeds mear fertrouwen krijst, dat dyn liif ek giet erfaren, oh hé, dy spanning fan dat momint, dat stressmomint fan dat ûngemak, dat is der net konstant.
Ja, sjoch dan soe ik sels alwer in dei nei wurk kinne en ja, sayts, dan krije je toch wer wat struktuer yn je leven.

Ja, en dat jout ek wer dy stress, jout dy stress ek wer romte, as je dat no net ha. Dus nee, dy stapkes wol ik wol, hoopje ik wol te setten. Ja, ik hoopje ek, ik hoopje dit jier dan eigentlik al.

Sjoch, ik, uh, no ja, frij let wekker, want dat sliepen dat, dat slagget altyd mar min. dus dat is no ja, meastal bin ik wat letter hear, dan binne de bern al it. Dan kom ik wat letter fan bêd ôf en dan, om tsien oere ofsa, gean ik wat langsum oan it wurk gewoan, no ja, kin alles fia de laptop dwaan. Dwaan. no, meastal tot tolve oere troch en no ja, ik moat mysels wol pauzes jaan en ja, dat doch ik net genôch. Uh, mar ja, dy konsintraasje, dat merk ik ek wol, dat, no ja, dat bliuwt ek noch wol in dinkje. Dan, no ja, fan tolve tot ien even pauze en dan meastal fan om ien oere noch even in healoerke ofsa. Dat is meastal hoe't myn dei der útsjocht en dan middeis, no ja, middeis sliep ik ek noch wol, no, ek noch wol geregeld. Uh, mar nee, sjoch, dêrnei is it wat, no ja, in protte binnen sit ik wol.
En is dat alle dagen deselde opbou sis mar? Of bist de iene dei om âlve oere en de oare dei om acht oere?
No, it is wol, it is wol frij, frij konsekwint dêryn, ja, ja. Wykeinen bin ik dan net oan it wurk, uh, mar ja, dan sit, no, it is ek net in protte wat je dwaan kinne dan.

Dus no ja, ergens hinne te gean of yn ieder gefal wer te wurkjen, ja, dat soe wol, ik hoopje dat dat in, no ja, ek wol in grut, no, miskien net oplosse kin mar wol, ja, as dat der wer is, dan kin ik wer dingen. Praat ik wer minsken, kin ik wer myn kollega's sjen. Ja, no ja. Ja, want no is it in bytsje, ik doch wol myn bêst, mar it fielt oan 'e ein fan 'e dei ek net as ik, ik fiel eigentlik, want oars hie ik dit yn in oerke dien wat ik no, no ja, de hiele dei doch. Dus it is ek in bytsje in teäterstikje soms fielt it wol.
As in teäterstikje?
Ja, dat ik dingen doch dy't, ik besykje it wol, mar ja, op papier, wat der allegear dien wurdt, dat is eigentlik niks. Nee.

Ja, it is net dat ik no oan 'e ein fan 'e dei de laptop ticht doch en tink fan wow, ik ha even wer wat delsetten. Nee, dat is zelden in kear miskien.
Ja. En wat docht dat mei dy dan?
Ja, ja. Ja, dat, ja. Ik wit wol, ik doch wol myn bêst en yn dat, yn dy sin bin ik ek wol, no, bin wol bliid mei wat ik doch. Mar, en inderdaad, se begripe it ek goed op it wurk hear, dat, no, dat, dêr krij ik wol goed gehoar fan.

Mar uh, nee, it is net sa dat ik no tink fan uh, ik bin myn baan echt goed oan it ferfoljen sa, ik doch wat ik kin, mar no, it wie net sa as earder.

En dan hiene je projekten, dan hiene je konferinsjes, oare dingen.

Ja, en dat fûn ik ek hiel moai mei iderien, ik koe altyd iderien. Ik, as ik yn it provinsjehûs troch it gebou rûn, ik prate mei iderien op 'e gong. Ja, en dan is it kofjeapparaat, ja, soksoart dingen. Ja, je belje af en toe noch wolris mei de minsken wêr't je in protte mei wienen, mar it is gewoan net itselde.
Nee, it is oars as je der binne as dat je thús sitte, dat is sa.
En ek al omdat je sa, omdat je wat minder wurk dogge, mar ik kollega's, want ja, je werke minder projekten, dus ja, dat, dat is ja, dat is wol ek noch wol in grut diel fan no ja, eventueel derby. Dat kin my ek wol wer stress jaan.

Ja. Dus en, mar ik hear dy ek sizzen, der is wol begryp ek fanút dyn wurk en fanút dyn omjouwing.

Ja. Ik bin hiel bliid dat ik myn famylje om my hinne ha.

Uh, boadskippen wurde faak troch de buorren wol dien. No ja, mei de bern is it wol in protte dingen tagelyk dus no, dêr wurdt in protte foar my soarge en dêr bin ik hiel bliid om. Uh, dus ús, ús leven ha we fierder wol. Mar goed noch. Ja, de bern ha der ek net ûnder te lijen. Uh, ja, behalve dan dat ik net, net de heit wêze kin dy't ik, no ja, wat ik altyd wie. En dat sjoch ik ek wol oan hun, dat fine sy lêstich. Dat sy ommers dan, no ja, as sy út skoalle komme en se komme mei dan tink ik, ja, ik bin sânentritich mar, ja, no ja, sânentritich fiel ik my op den duer net altiten hear, dat is hiel oars.
Nee, want hoe âld binne dyn bern?
Ja, de iene is acht en de oare is no, is no fiif.
Ja, se binne ek jong noch, hè.
Ja, jong. En in protte, wol in protte dwaan, wy giene doe't ik, froeger wol op paad, fytse en nei de bosk ta, dat, ja, bosk soe eventueel noch kinne. Mar ik kin der net oan tinke om mei dy bern op 'e fyts te sitten, nee.
Wy ha wol in moai boekje datst meinimme kinst, dy't ek geskikt binne foar dyn bern, om te lêzen fan goh, watfoar klachten, wêr hat heit lêst fan?

Dat it jo in bytsje helpt om it by hun ek in bytsje.

Ja. Dus nee, dat, of as se miskien in kear even delkomme kinne ofsa, no ja, dat se yts derfan meikrije kinne, want it is foar hun no ek, ja, sy fûnen it altyd lêstich om ek thús mar net oer te praten, want ja, dan sjogge se wol yn 'e eagen fan ja, ik bin net mear sa as ik wie. Dus no ja, dat sy dêr in bytsje begryp en dêr ek yn meigroeie kinne.
Ja, en foar dyn frou miskien ek, hè. Ja.

Ja. Dat, ja, sayts, dêr soe ik ek wol seker foar iepen stean, ja. Oké.

Ja, wy kinne noch wol even trochgean hear.
Hé, we ha no in hiel soad dingen besprutsen en dien en do hast dyn huidige situaasje ferteld, soest wol hiel graach wolle, wat stikken fan dyn leven wer werom hawwe wolle. Hoe soest eigentlik wolle dat dyn situaasje der oer in pear moanne útsjoch?
Ja, myn ideaalbyld is dat ik it allegear wer wat oppakke kin. It hoecht ek net allegear yn ien kear want ik sjoch dat ek wol, dat is, no, dan oerrin ik mysels, dat wurdt fierste folle. Mar ja, as ik langsumoan, no ja, in blokje om dwaan kin mei de bern, miskien sels nei skoalle bringe, soksoarte dingen, uh, en noch in kear nei it wurk ta. Dus no ja, ik hoopje gewoan langsum in bytsje dy stappen te setten. En ik tink ek wol fan as ik ien kear dêrmei begûn bin, dan tink ik ek wol dat it wol, no ja, it wie sa no en dan in hiele berch om op te klimmen, mar as ik ien kear in bytsje begûn bin mei de dingen, dan hoopje ik ek dat dy elkoar wol fersterkje, fersterkje kinne. In kear, je kinne der ek wol enerzjy fan krije, om dy nije dingen te dwaan en dat it goed giet.
Oh, dat sjochst, dat sjochst wol, hè, fan dat dat wat opleverje kin. En wat soest nedich hawwe om dan in earste lytse stapke sette te kinnen?
Ja, toch wol in bytsje uh, support. In bytsje minsken, no, yn ieder gefal dat ik ergens op wer weromfalle kin. Want as ik no bijvoorbeeld nei it wurk gean soe, dan kin dat, no ja, dan sjoch ik allegear bearen op 'e wei om it sa mar te sizzen. Uh, dus no ja, miskien moat ik dêr dan ek wol, no ja, miskien noch iepener yn wêze. Fan ja, ik moat wol, as der wat is, wol ik wol graach minsken om my hinne ha, dy't my, no, yn it erchste gefal aanst nei hûs ta bringe kinne. Dus, nee, dat wol echt, it fertrouwen tsjinoer dy minsken, tsjinoer elkoar, mar ek tsjinoer mysels. Af en toe ha ik dy eangst foar dat it komt.
Ja, de eangst foar de eangst.
Eangst foar de eangst. Uh, dat is faak binne je te bang idee, uh, dat ek noch wol fuort te heljen want no ja, it hoecht, meastal gebeurt it net. Mar it feit dat je tinke dat it gebeure kin, dan kin it yn ien kear oeral wêze. En dat makket it eigentlik folle grutter dan it is.

Dus dat, dat, no ja, dêr sjoch ik wol, dêr sjoch ik wol de kearn fan it probleem ek wol gruttendiels wei kommen.
Hé, en hast alris besocht om, ik hear dy krekt sizzen, hè, mei myn bern in lyts blokje om ofsa. Hast alris besocht om dat te dwaan yn in omjouwing wêr't bijvoorbeeld net safolle ferkear is? Om even uh.

En dat dogge we ek wol mear no. Dus yn dy sin sjoch ik wol, no ja, ien fan de lytse ferbetteringen fan de lêste maand, dat we dat bijvoorbeeld wol. No, sjoch, ik wol dat sy dat ek allegear moai fine, dat ik toch wer wat, no ja, mobiler wurd, dat ik toch wer wat mear derop út bin. Uh, en dan is it mar in lyts rûntsje soms hear, mar dan, ja, ha je toch even wat, toch even wat by d'ein hân.

Ja, dat kin hiel ferskillend wêze. Want it kin, it kin hiel moai wêze en dan, no ja, dan is it even hielendal fuort, mar it kin ek wêze dat, no ja, dat it wol wat opkomt. It, no ja, meastal giet it wol goed. Mar ja, as je dan krekt wol wer in oar slachje dogge en je komme wol wer yn it ferkear of je komme, no ja, dêr komt wol, wat is it, in motor of wat dan ek mar del, dan kin dat ek yn ien kear wer hiel oars gean. Dan kin it der yn ien kear wer ynsjitte. Ja. Ja. Ja, mar ik sjoch oan 'e oare kant ek wol dat dêr, no ja, dat is ek alwer oars as in pear maand lyn.

Mar der sit wol wat fan feroaring yn.
Ja, dan binne it mar lytse dinkjes, mar ja, dat soene je wol sizze kinne ja. Dat der dêryn wol uh, no krekt wat better wurdt, ja.
Hé, en we ha no wol sakrekt besocht om it yn kaart te bringen, fan wat binne no de klachten dy'tst hast en dy'tst fielst yn dyn liif en yn dyn holle, hè. Uh, myn foarstel soe wêze dat ik dy wat ynformaasjeboekjes meijou en dat we in nije ôfspraak meitsje om dan samen even echt nei in plan te gean. Uh, mar hoe soe it foar dy wêze om yn dy tuskenlizzende tiid, hè, tusken no en de ôfspraak dy't noch kommen giet, uh, om uh, toch ris te oefenjen mei in lyts útstapke nei it park sa'tst al seist, hè, dat we dat toch in bytsje faker gean dwaan yn dy tuskenlizzende perioade?
Oké. Dus dan soest eigentlik as earste stap al sizze fan oh, probearje dat nochris.

Ja, twa kear sjoch ik noch wol sitten. Dat, dat kin ik noch wol, kin ik noch wol oan, ja.
En dan wol ik dy ek freegje om dan foar dysels uh, ast wer weromkomst, fan hoe is dit no gien? Hè, wat is der no gebeurd? Om eigentlik wat dyn frou sei, hè, toch in bytsje, watfoar dingen triggerje dat no sis mar, dat we dêr dan hiel foarsichtich dat in bytsje yn kaart gean bringen.
No ja, dat we in bytsje, no ja, wat sicht op krije? Of wat wolst dan?
Ja, presys dat en datst foar dysels opskriuwst, mar wat erfaar ik dan yn myn liif? Wat gebeurt der dan op dat momint? En hoe gau bin ik dat wer kwyt as ik thús bin?

Dat we dêr noch in bytsje mear byld bij krijen gean.
Ja. Ja. Ja, ik merk sels ek wol, as ik dan even bûten west bin, dan giet it, dan geane oare dingen, kinne ek alwer wat better gean, dat sliepen en no ja, thús dingen dwaan, iten meitsje en oare dingen, dat, no ja, dat. Dus dêr sjoch ik wol, no, dêr sjoch ik wol nei út om sokke dingen mear te dwaan.
En we ha it hân oer, hè, do hiest fragen oer soe ik ek medisinen brûke kinne? Hè, foar it sliepen of om dy skerpe rantsjes fan dy eangst fuort te heljen. Uh, ik ha ek sein, dat kin allinnich, hè, dat kin yn gearwurking mei in, mei in dokter. Uh, dêr kinst ek in ôfspraak foar meitsje fan goh, ik ha no in pear kear nei in psycholooch west en hjir ha we it oer hân, wat binne de mooglikheden en hoe sjocht de dokter dat foar dy?
Ja, en soesto dat dan trochjaan kinne of moat ik dan noch in kear dan delkomme?
Hoechst net, do moatst mei dyn eigen húsarts even gewoan wêze, mar ik kin dan wol even in briefke foar skriuwe wat wy bepraat hawwe, sadat dy dat helpt yn it petear mei de húsdokter.
Ja. Ja, en watfoar termyn tinkst dat of stean dêr ek wachttiden foar?
Foar de uh, dat hinget fan dyn húsdokter ôf, hoe drok oft dy it hat fansels, mar dêr kinst hjoed belje foar in ôfspraak, dan kinst fêst dizze wike noch telâne derfoar.
Oké, dus dan ik gewoan, no ja, soene we dêr dus al frij gau nei sjen kinne.

Oké, ja, dat soe ek wol yts wêze dêr't ik wol, no, dêr bin ik ek wol, stean ik ek wol iepen foar, om dat ris te besykjen.

Ja, no, is ek sa. En uh, de folders foar de EMDR en de kognitive terapy krijst dan mei. En ferdjipje dy dêr even yn en dan de folgjende kear dat we mekoar sjogge, meitsje we in keuze fan uh.

Welke kant gean we op? Hè, dan kinst earst even alles rêstich neilêze, mei dyn frou even besjen miskien.
En hiest dat foar myn bern ek noch?
Ha ik ek in boekje, dy jou ik mei dy mei.

En dan meitsje we yn it ferfolch in ôfspraak, meitsje we dêr in moai plan fan oanpak foar en dan uh, meitsje we fuort ek de ôfspraken, want ik moat moandeis datst ek al witst fan hé, wannear komt wat. Uh, dat helpt ek in bytsje yn dy struktuer.
Ja, ha je yts om ek in bytsje nei út te sjen.

Dit, dit kin wol. Ja, nee, ik bin no ja, ik bin der hiel bliid mei dat we hjirmei begjinne kinne en dat hie ik in pear moanne lyn, no, hat myn frou it ek sein fan ja, we kinne it wolris besykje, mar dan hiene we ek sels wat in ôfspraak ynpland, mar nee, hinne gean koe ik net. Dus ik bin wol hiel bliid dat ik, no ja, dêr ek wer de lytse stapkes better yn wurde kin. Dus uh, nee, ik bin hiel bliid dat, no ja, dat we dit toch in protte dingen wol in plakje jaan kinne. En dat der eventueel wol uitzicht is ek op verbetering, dus ja.
Hasto oars noch fragen oer de dingen dy't we besprutsen hawwe?
Uh, ja, ik.
Of oer wat noch kommen giet?

Nee, seker net.
En dan, dan wit ik ek dat ik, no ja, by jim ek wol terjochte kin.

Dus dêr bin ik wol hiel bliid mei, omdat, ja, dat stikje heard te hawwen.

Wol mei spanning, ja, ja, ik merk wol uh, sjoch, it fielt ek wol wat, it is ek oars as mei minsken prate dy't ik ken, want sjoch, dy ha it ek meimakke dat ik yn koma lein ha, uh, dus dy sjogge der ek oars nei. Dy witte ek hoe't it thús, watfoar ympakt it hat, hat hân, dus, hân hat, uh, dus uh, nee, ik fyn it wol, om der eigentlik, ja, om dat hielendal wer op te bouwen fanôf ien, mei ien dy't dêr, ja, bûten stiet, dat hat wol hiel, no, dat fielt wol, dat is wol in nij gefoel om it sa mar te sizzen.

Ja, en dat jout oan 'e iene kant ek wol mear rêst as ik tocht hie. As der toch ien is dy't it goed snapt en no ja, wêr't ik earder ek al mei wurke ha, dus dat, dêr bin ik bliid om.
No, hartstikke moai.
Ja, dus uh, no ja, dan sjoch ik út nei, nei it trajekt. Ja.
Bêst genôch. Ik pak de spullen even foar dy en dan meitsje we fuort even in ôfspraak foar de folgjende kear.
Ja, no, it is ek presys tolve oere, dus uh.
Oh, bêst genôch.